Dankjewol.
No, ik ha wat begrepen, dat jo klachten ha fan hertkloppingen. Kinne jo dêr yts mear oer fertelle?
Ja, no, ik ha al in oantal wiken dat ik sa no en dan, no, net lekker bin en dan giet it hert tekear en dan wurd ik wat switterich en dan tink ik no, wat is der no? Dus ja, en toen sei myn mem op in gegeven momint, ik fyn toch datst even hinne gean moatst. Dus no ja, dus ik tink, ik moat toch mar even in ôfspraak meitsje.
Ja. Ja. No, helemaal goed. En uh, sinds wannear hast dêr lêst fan?
Dat is no al in pear, dat is al eventsjes, mar it is sa no en dan.

Ja. Ja, trije maand ofsa. Ja.
Oké. En uh, de klachten binne dus wat hertkloppingen, wat switterich wurde, gewoan net lekker dan?
Nee, nee.
Oké. En uh, is der ek in bepaald momint wannear'tst dêr foaral lêst fan krijst? Datst seist, as ik my drok meitsje of as ik te sporten gean of gewoan yn rêst kin it ek?
Uh, no, ik tink wol dat it foaral by it oereinkommen is en yn beweging komme, dat it toch uh, dat it my dan oerkomt.

Oké. En uh, is der yn 'e ôfrûne trije maand, is der ek noch yts oars yn dyn leven wurden? Datst ekstra stress hast bijvoorbeeld? Of dat der yts is gebeurd? Of?
No ja, ja, ik bin te studearjen gien. Is dat uh, ja, it is wol wat feroare fansels, mar om no te sizzen dat ik der in hiel soad stress fan ha. Nee, it is foaral allegear hiel leuk en ûntdekke.
Ja, presys. Oké. En mei dat ûntdekken, is dêr ek wolris datst no roken gien bist of folle alkohol drinkst? Of falt it allegear ta?
Nee, roke doch ik net, en alkohol, ja, no ja, ik nim wolris ien, mar ik bin noait dronken, of nee. Net sa faak, allinnich ja, as we de stêd even yngean, dan nim ik ek even ientsje.
Ja, oké. En uh, hast fierder ek noch ergens oare klachten fan? Of ergens lêst fan?

Oké. En uh, by dat oereinkommen, hè, ast dy klachten dan krijst, hast ek wolris hân datst út 'e tiid rekke bist? Of dat net? Of miskien datst tochtst datst út 'e tiid gean soest?

En even dyn hertslach. En uh, dat wol ik even in pear kear dwaan. Dus ik wol it ek, hè, ast sitst dwaan en dan wol ik it dan op it momint datst stean giest.

En ast wat langer stiest, doch ik it noch in kear. Dus uh, dy trije kear gean we no even dwaan. Meie jo earst gewoan rêstich sitten gean, fuotten neist elkoar, relax. En dan doch ik de bân om en dy giet oppompen en dan kin ik dêrmei de bloeddruk mjitte. Oké. Dan meist no stean gean, dan dogge we itselde noch in kear.

Oh ja, sorry, ik sil niks sizze.
Oké, en dan wachtsje we eventsjes en dan doch ik him sa noch in kear, ast wat langer stiest. Oké, no, wat ik sjoch is dat dyn bloeddruk op sich bêst wol netsjes is, hè, ik hie eigentlik ek net oars ferwachte by iemand fan dyn leeftiid, mar asto hiel rêstich sitst, dan is dyn hertslach, no, rûn de tachtich en ast dan stean giest, dan springt dy ynienen omheech nei hûndertfjirtich. En dat is bêst wol hurd. Dat is bêst wol rap. Uh.
En dêr kinne dy klachten dan ek fan komme?
Ja, dat tink ik wol, ja. Uh, no is it goed, hè, om even in ôfspraak by de kardiolooch te meitsjen, dy kin wat uitgebreider ûndersyk dwaan. Dy kin dêr ek wat mear oer fertelle as dat ik dat kin, mar ik kin my hiel bot foarstelle dat, omdat dat hert ynienen fan rêst nei hartstikke hurde aksje giet, datst dêr net sa lekker fan wurdst.
Oké. En hoe kin soks dan, muoilike fraach? Uh. Ik sjoch soms ek wol dat se dan thuisarts.nl derby pakke, mar stiet soks dêr ek op, tinke je?
No, dat soe hiel goed kinne. Ik sjoch it eigentlik net op thuisarts stean. It is folgens my ek net, it is net in aandoening dy't al hiel lang bekend is, wêr't hiel folle ûndersyk nei dien is. Uh, oké. Wat, ja, wat eigentlik, dat neame we dan POTS, ast dat hast, dat stiet foar posturaal orthostatisch tachycardie syndroom, hiel muoilik wurd, komt der eigentlik op del, dat op it momint datst stean giest, dat dyn hertslach omheech giet. En dat hat te meitsjen mei normaal, ast dan stean giest, dan reagearret dyn lichem derop, want de zwaartekracht wurket en oars soe al dyn bloed nei beneden sakje. Dat wolle dyn hersenen net, dus dy bloedfaten, dy knipe samen. Ast POTS hast, dan reagearje dyn bloedfaten net helemaal goed op it sinjaal om samen te knipen. Hjirtroch giet it bloed nei it ûnderste diel fan dyn lichem en tinkt dyn lichem, shit, ik moat oan it wurk, en dy giet de hertslach opfieren, sadat it bloed asnoch omheech pompt wurdt.

Uh, hè, yn earste ynstânsje, omdat der te min bloed by de hersenen komt, uh, fielst dy wat draaierich, wat dûzelich, net helemaal lekker. En uh, der komme wat hormoanen frij, dy't derfoar soargje dat de hertslach omheech giet en trochdat de hertslach omheech giet, kinst dy ek wat gejaagd fiele, wat, hè, wat opgejaagd, wat senuwachtich. Uh, en dêr kinst bijvoorbeeld draaierich fan wurde, dûzelich, miskien sels wol út 'e tiid gean. Uh, soms wurde minsken ek ljocht yn 'e holle, of dat se mislik wurde derfan. Uh, ja, dat in bytsje.
Ja, ik bin ek wolris beroerd inderdaad, dan, dus dat soe wol derby pasje kinne dus. Ja, oké. No. No, dan wit ik yn ieder gefal dat it dêr miskien mei te meitsjen hat.

En jo seinen dat it dan ferstannich is om nei de kardiolooch te gean.
Ja, ik gean even oerlizzen mei de kardiolooch, dy ropt jo dan op foar in ôfspraak om even fierder ûndersyk te dwaan. Dy hat wat akkuratere mjitynstruminten, dy kin dan goed de hertslach sjen. Dat testje sil der ûngefear itselde útsjen as wat ik die, mar ja. Ja, en dy kin dan ek fierder mei jo beprate wat de goeie stappen binne, want dat soe.
Want kinne je dan medisinen slikke? Ja, dat witte jo miskien net, dat moat de kardiolooch miskien fertelle.
Ja. Ja, ik tink dat it wol kin, datst miskien, hè, in hertslachferleger krijst. Mar ja, dat is yts wêr't we goed oer neitinke moatte, want do bist noch sa jong. Kinst ek net dyn hiele leven oan de pillen sitte. Dus, uh.

Nee, dat snap ik. Mar miskien in bêtablokker, dat dat yn elts gefal ter overbrugging wol even noflik is, want it is echt net om elke kear ast opstiest dy sa ferfelend te fielen.
Nee, nee, kloppet, dit is ek net noflik, nee, nee. Oké, no, dankjewol foar de útlis en uh, ik wachtsje even ôf wat der út it oerlis fan de kardiolooch komt.
Goed, dan hâld ik jo op 'e hichte.